Petear twa.
Goeiemoarn, ik bin húsarts. Wêr komme jo foar?
Goeiemoarn, no myn longen dy dogge hartstikke sear. Ik ha al fiif dagen lêst en mei sykheljen en dat soart saken. Dus ik tink mar even lâns de húsarts.

Ja, it is by it sykheljen, elke kear as ik yn of útademje en dan lûkt it sa en dan drukt it sa en dat is gewoan, ja, dat docht hartstikke sear. En it stekt in bytsje.

Ja, in bytsje yn 'e midden, ik tink in bytsje links foaral wat. Mar ja, dy stekken dy komme oeral in bytsje wei. Dus ja.
En sinds fiif dagen sizze jo. En moatte je dêr ek by hoastje?

En hoastje jo ek slimen op?
Ja, somtiden, as ik moarns wekker wurd, dan ha ik dêr wolris lêst fan, ja.
En binne dy grien of wyt of trochsichtich?
Dy binne grien.
En ha jo der ek oare klachten by, dat jo benaud binne, achter de pûst?
No dat falt my op sich wol wat ta, want ik rin wol in soad, ik draaf wol in soad, en nee, it is foaral dat it dan stekt en lûkt en dat soart saken, mar benaudens, dat falt my eins bêst noch wol ta.

Nee, eins net. Nee, want ik rook wolris sjekjes en dat soart saken, dus dat is miskien net hiel erch tûk, mar foar de rest, om no te sizzen, nee.
En hoefolle sjekjes roke jo per dei?

In heale pûde. En ek wol sigaretten?
Nee, nee, dêr bin ik net sa fan.
Nee. En hoefolle jier roke jo?
No, ik tink no in jier as sân, acht.
Ja. En dat hoastjen, ha jo dat wolris faker? Ha ja dit wolris faker hân?
Nee, dit is eins foar it earst. Ja, je ha wolris in kear yts fan in grypke of sokyts, mar it is no echt dat it stekt en lûkt en alles, dat is toch wol, ja, oars.

Dat is ek alwer in dik healjier lyn. Ja. Toen hie ik der noch gjin lêst fan.

Nee, wat ik sis, ik bin wolris oan it rinnen, oan it draven, as ik it dan hiel mâl ha dien, dan ha ik der wolris in lyts bytsje lêst fan, mar dat falt my eins altyd wol wat mei.
Mar net dikke, reade kûten?
Nee, dat falt my eins wol wat ta.

Ja, folgens my ha ik noch ergens noch yts fan in achteromke en dêr ha ik ek wolris wat heard, dat it dêr mei de longen wolris wat minder wie, mar wat it no krekt wie, nee, dat wit ik eins ek net mear.

Poeh. Dat soe ik net witte, nee. Ja, ergens ha ik wolris yts heard fan in tia of in hersenbloeding, ik ha wolris heard dat it mei stollingen, no ja, yts yn dy rjochting soe kinne wêze, mar nee.

Dêr ha ik noch noait fan heard, nee.
Goed. En wat is presys jo fraach oan my?
No ja, ik ha dus lêst fan myn longen en ik soe graach better wolle wurde, dus ja, as jo dêr yts foar hawwe, of wat tips of wat medisinen of wat dan ek, dat soe wol moai wêze.

Ja, ik lêst ek wol in gleske.
Ja. En drinke jo elke dei?
No, meastal rûn de wykeinen, benammen, ja.
Ja. En wat drinke jo dan?

En yts sterkers is dan?
Ja, yts fan in wodka of in Goldstrike of ja, gewoan wat fan dat soart spul, no, wat shotsjes.

Ja, in bearenburchje, hearlik, hearlik, hearlik.
Ja. En hoefolle glêzen drinke jo dan yn it wykein?
Ja, soms dan is it freed en dan tink ik nei ien, ja ik fyn it eins wol wer bêst west. Mar soms, ja, dan ha je toch wer in feestje en dan gean der toch wol, no ja, in stik as tolve. Ja.
Ja, dus jo sitte eins op freed, sneon, snein gemiddeld?
Ja, dat is gemiddeld wol in stik as wat op in dei. Ja.

Nee, nee, dêr ha ik it net sa op, nee.
Uh, dan gean we no oan it lichaamlik ûndersyk, dan woe ik je even ûndersykje. Dus dan meie je wol even de bovenklean útdwaan, dus even de blûze út en dat it liif bleat wurdt. Ja, dan pak ik de stetoskoop. Ik moat der even wat ynkomme hear, mar. Uh. Je meie even djip yn en útademje, mei de mûle iepen. Ja, en ik sis dit noait lûdop, dus even skeakelje hear.
Ja, dat is bêst hear.
No, wat ik hear, binne wat pipende en brommende gelûden. En ik hear ûnderoan wat kreakjen. Dat neame we krepitaasjes en wat brommende en pipende rhonchi. Ja, it klinkt asof jo toch in longûntstekking ha.
Oei, wat in muoilike wurden allegear. Ja, it oerkomt je.
Ja, ik sil it even útlizze. Want, ja, in longûntstekking dat kin wol ûntstean. No, ik gean noch even werom op it lichaamlik ûndersyk, want ik ha noch net alles dien.

Mar ik doch even in kniperke om jo finger, dan mjit ik de saturaasje even, dat is it soerstofgehalte yn it bloed. No, dat sjocht der goed út, dat is sânennjoggentich prosint en in hertslach fan hûnderttolve, dus dy is wol wat te snel. No, dan mjitte we noch even de temperatuer yn jo ear. No, jo ha toch wol wat koarts, achtentritich heal.
Oei, dat is net sa moai.
Nee, dus it liket der toch op dat je in longûntstekking ha. Uh, en ja, dat binne muoilike wurden, ja hè, faak begjint dat mei in firusynfeksje, dat je toch wat ferkâlden binne of wat griperich en dan kin der in bakteriële ynfeksje oerhinne komme. En dat giet dan djipper yn 'e longen, giet dat sich ûntwikkeljen. En dan sitte der toch faak wat bakteriën dy't jo dy hoastklachten jouwe, en dat sike gefoel en dy pine.
Ja, op sa'n manier. Ja, ja. Dat is net sa moai om te hearren.

Mar in firus, dus. Dus fan it roken komt it net?
No, it roken helpt net mei dêryn.

Wat úteinlik, as je hiel lang roken bliuwe. En ik wit net, roke je swiere sjek of de milde sjek?
Ja, de milde sjekjes, mar dan moat ik no mar in kear stopje, bin ik bang.
Ja, stopje is altyd goed. En altyd goed op elke leeftiid, hè, want it jout toch wer herstel fan 'e longen, en as je roke, dan kin de elastisiteit fan 'e longblaaskes ek achterútgean, en dan kin op in gegeven momint de rek derút gean, en dan kinne je lêst krije fan syktes as COPD.
Ja, dat moatte we net ha fansels, nee, nee.
En ik wit ek net oft der astma yn jo famylje foarkomt?
No, gjin idee. No moat ik sizze dat, ja, myn âlders, dy wiene noait hiel erch sportyf en dan seine we it wolris, mar oft it no ek echt astma wie, dat gjin idee.

Ikke noch noait, nee, nee.
Nee, dy pufkes dy binne der dan foar, hè, by astma, om de luchtwegen wat wider iepen te setten, sadatst wat mear lucht krijst, en der binne ek ûntstekkingsremmende medikaasje. Dus as jo faker longûntstekking ûntwikkelje en jo bliuwe toch wat klachten hâlde, dan kinne we altyd sokke pufkes ris in kear probearje.
Ja, presys, ja. Want dit is no foar it earst, dus dat skeelt gelokkich, mar nee, ik hoopje ek net dat ik it faker krij natuerlik.
Nee, seker net. Ja. En stopje mei roke, dat kinne wy jo oanbiede fia de praktykûndersteuner, hè, dat is ien dy't jo begeliede kin mei it stopjen mei roken.

Ja, dêr binne medisinen foar, hè. Nikotinepleisters, of nikotinekaugom, mar der binne ek oare medisinen, dy't de hang nei de nikotine wat ôfnimme litte kinne.
Ja, sa. En wat kostet dat dan?

Oh, no ja, dan moatte we dat mar in kear besykje.
Dus eigentlik alle soarch hjir yn 'e húsartsesoarch, dat wurdt fergoede. Hè, soms moatte je wat bybetelje foar medisinen, mar dat is it moaiste oan de earste lijn, dat komt allegear út it basispakket.
Oh, geweldich. Wat in service.

Ja, ja, no ja, dan moatte we dêr mar in grap fan ha.
Ja, no ik hear dat jo wol motivearre binne om te stopjen mei roken.
Ja, seker, seker, dat moatte je net te folle dwaan, hè. Dus, nee. Nee, en dy pine, dat is dan toch wol in, ja, hoe seist dat, toch wol in trigger om te sizzen dan moat it no mar ris in kear wêze, hè, dan moat it no mar in kear heve.
Ja, foar dy pine, hè, kinne je eventueel noch parasetamol nimme, trije tot fjouwer kear deis tûzen milligram, hè, dat binne twa tabletsjes. Twa tabletsjes tagelyk wurket better dan ien tabletsje.
Oké, oké.

Ja, want soms dan stekt it wol echt hiel erch. Mei ik der dan ek trije nimme, of is dat dan wer oei?
Nee, trije is net goed, want it kin leverproblemen jaan, en by parasetamol is it eigentlik hiel moai, dat je kinne hiel lang fjouwer kear deis twa nimme, mar as je mear nimme, dan kinne je hiel snel leverproblemen krije. En dat hâldt eigentlik leverfergiftiging yn.
Ja, want dat ha we dan wol wer in soad by ús thús allegear. Hè, no ja, slechte levers en dat soart saken. Dus dêr meitsje ik my noch wol in bytsje soargen oer.
Ja, ja. Ik woe noch even wer werom op dy longen, dan kom ik sa noch even wer werom op dy lever.

Uh, want, hè, dy stekkende pine, je binne gelokkich net benaud, mar uh, pine kin ek wêze by longemboly. Dus ik wit net, sit de pine ek fêst oan it ademjen?
Ja, as ik sykhelje, dan is de pine wol erger, ja, dat merk ik wol, ja.
Ja. Hè, dus neist dy antybioatikumkuer wol ik toch ek dan even wat bloed prikke litte, hè, om te sjen oft dêr miskien toch in emboly noch sit.

Hè, dan prikke we even wat bloed, en dan krije je hjoed ek de útslach.

Ja, dat moat even yn it priklaboratoarium, hè, dat kin ik yn it sikehûs, dat kin yn 'e húsartsepraktyk. Hè, dat kin by ús oan 'e baly, dêr kinne jo in ôfspraak meitsje, bijvoorbeeld. Hè, mar dan belje ik wol even de assistinte, want dat moat hjoed wol even gebeure dan.

Hè, en as dy ferhege is, dan moatte je wol nei it sikehûs foar fierder ûndersyk om te sjen oft der inderdaad in longemboly sit of net.
Ik ha 'm yn 'e gaten. Ja, nee, dan gean ik sa even by de baly del, dan meitsje ik drekst even in ôfspraak, ja.

Ja, sjoch, dy sjekjes en dat alkohol, sjoch, it is no foaral yn 'e wykeinen, mar dêrfoar wie it wolris ytsjes mear. Dus miskien dat it ek wol in bytsje oan ússels leit, mar ja, dat witte je net, hè.
Ha je sels ek noch búkklachten dêrby dan?
No, nee, net spesifyk, it is foaral by ús âlders en dat soart saken wat. It skynt dat wy leverklachten hawwe.
En is it dan leversteatoaze, leverferfetting, leversirroaze, leverkanker, hepatitis?

Ja. Ha jo noch fragen?
Nee, fierder eins net, nee, dat wie it wol.
Ja, no, antybioatika, dat is dan amoxicilline, woe ik foarskriuwe. En dat meie je trije kear deis mei in tablet nimme. En dan moatte je eigentlik nei twa dagen wol ferbettering merke. As je nei twa dagen tinke fan ja dit giet de ferkearde kant op, je wurde siker, je krije koarts, je wurde benaud of je sizze fan no dit helpt echt helemaal niks, kom dan asjebleaft wer werom. Dan ûndersykje ik jo noch in kear en dan moatte we even sjen oft we it oars behannelje kinne.

Hè, we litte ek wolris in foto meitsje, hè, as it hoastjen langer as seis wiken duorret. Hè, seis wiken, dat mei nei in ynfeksje. Dus je meie noch best wol lang hoastklachten hâlde. Mar as it langer duorret, ja, dan kinne we der ek foar kieze om in röntgenfoto te meitsjen.

Ja, no, dan stjoer ik jo ek nei it sikehûs, meitsje se dêr in röntgenfoto fan 'e longen. En dan kinne we sjen oft dêr in ontsteking sit of yts oars.
Ja, super. No ja, dan witte je teminsten wat it is, no. Dus dan mar ytsjes mear testen en scans. No ja, ik hear krekt dat it allegear net al te djoer is, dus wat dat betreft. Of dizze wol wer? Oh ja.
No ja, it eigen risiko, dat giet mei it ferwizen nei it sikehûs, dan moatte je wol wat bybetelje. En dat is dan it eigen risiko, hè, en as dat op is, dan wurdt dat fierder ek wer fergoede.

Ja, je binne goed fersekere?
Ja, ja.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

Nou, nee, eins net, nee, nee.
Nee. En oare medisinen?
No ja, aspiryntsjes, dat soart dingen, ja, as ik ris in kear ergens lêst fan ha, ja, yts fan in parasetamoltsje wol. Mar ik hear krekt, net mear as twa tagelikertiid, dus dan hâlde we it dêr moai by.
Ja. Jo ha wolris wat mear nommen?
Ja, no ja, as it dan wat stekt of wat oare gekke dinkjes, dan ha je wolris ergens lêst fan no, dus dan even in piltsje deryn.
Oh, no, witte je wat, ik prik dan op de d-dimeren, mar dan prik ik ek wol even op 'e leverwaardes en noch op bloedearmoede en ontstekingswaardes nim ik ek even mei. Hè, dat binne in pear buiskes, dat is mar ien prik, mar dan ha we wol fuort in folledich byld.
No, dat soe super wêze. Super, dan dogge we dat.